Goeiemiddei, jo prate mei menear De Boer fan Koudum.

Uh, ja, ik belje even, want ik ha lêst fan 'e earm. Ik ha in soad pine oan 'e bûtenkant fan 'e earmtakke en uh, ja, dy pine dy wurdt slimmer as ik, as ik myn earm optil en strielt ek út nei de rêst fan de earm, benammen nei boppe ta. Uh, ja, de pine sit allinnich oan 'e rjochterkant, ik bin ek rjochtshandich. Dus ik wit net oft dat dêrmei te krijen hawwe kin.
Ja, dus dy earm brûkst in protte.

Uh, ja, de pine is der sûnt in pear wiken en uh, ja, ik sliep der ek min fan. Elke kear as ik nachts omdraai, sis mar op myn rjochterearm draai, dan uh.

Dan wurd ik der echt wekker fan. Dus it is echt slim, ik tocht earst, ik sjoch it even oan. Even sjen oft it, no, oft it fan himsels wer oergiet. En ik nim wol parasetamoltsjes ensa, want ik tink, no ja, goed, as je dokter net hoege te beljen, dan doch ik it net. Mar it wurdt no toch wol sa slim dat ik tink no, ik moat mar even sjen oft der wat oan dien wurde kin.

Want sa, sa kin it net mear.
Nee, want ast de earm brûkst, hè, foaral mei tillen, hast dan it measte lêst?

Mei ynspanning, ja.

Ynspanne, ek gewoan as ik de earm al überhaupt optil, dan fernim ik it al.
Mar fielst it dan yn dyn, yn dyn ûnderearm?
Ja, oan 'e bûtenkant fan 'e earmtakke.
Oan 'e earm, oké. Ja.

En dan strielt it helemaal tot oan de skouder ta, fielst it.
Ja, ja. Ek in lyts bytsje nei ûnderen, mar benammen nei boppe ta.

Ja. En is er ek waarm? Want dat wol dan ek wolris.

Ja, ja. Net dik?
In lyts bytsje.

Ja, dêr wie ik ek al wat bang foar.
Ja. Uh, no wie ik der even ôf. No moat ik even sjen. Uh, en do hiest as wurk? Sitst in protte mei de kompjûter?

Och, ja. Dus do moatst in protte sjorre en lûke.
Ja, it is dreech wurk en ek mei de kroade sjouwe.
Ja, ja. Dat is swier wurk.
Ja, dat is it ek. Dus ik bin der no sûnt in pear dagen ek út.

Mar ja, dat koe net mear, want it die sa'n sear.
Ja. No, it klinkt inderdaad oftsto wat in ontsteking yn dyn earm hast. En uh, wat we dan wolris dogge, is dat we even in kuerke jouwe yn 'e foarm fan pynstilling en ontstekingremmer. Ik wit net oftst dêr wolris fan heard hast?

Nee, no, dat is dan tink ik wol ferstannich, dat we dêrmei begjinne. Mar ik gean dit even mei de húsarts oerlizzen en ik set dyn ferhaaltsje even út nei him ta en dan tink ik wol datst dêr even wat foar krijst, yn 'e foarm fan in tabletsje. En faak is dat diclofenac wat we dan wol jouwe. Hast wol in sterke mage? Of hast ek snel lêst fan?

Dat is wol oké. Goedzo. No, dan soest dêr eigentlik trije kear per dei ien fan nimme moatte en sa nedich, as dat noch net voldoende helpt, meist dêr ek noch fjouwer kear deis twa parasetamol byslikke.
En moat ik dan dy by jim ophelje? Of hoe wurket dat?

En dan is dat der hjoed al?
Ja hear, ja. Kinst ein fan 'e middei tusken healwei fjouweren en healwei seizen, leit dat wol klear. En dan begjinst dêrmei en sa nedich dochst noch parasetamol derby. De fysioterapeut is ek noch in hiel goed yts, om dy even te beljen. Want dy kin dat faak toch mei oefeningen enzovoort, hè, ek noch hiel folle ferbetterje.
Jo tinke wol dat der ek oefeningen, dat dat wol helpe kin?
Ja, ja, seker witte. En wurk, ja, ik mei natuerlik net advisearje om net te wurkjen, mar ik soe toch even of oanpasse, of even rêst nimme inderdaad. Want oars bin ik bang datst straks noch folle mear lêst krijst.
Dêr sil de baas net sa bliid mei wêze tink ik, mar ja. Ik tink as ik no trochwurkje, dan lis ik der miskien noch wol folle langer út.

Mei de diclofenac.
Ja, en as dat net sa is, dan moatst ús even wer belje, want dan moatst mar even langskomme. Dan moat dokter earst mar even nei de earm sjen.

Dêr gean we wol fanút. Mar dan moatst it dus wol ek wat rêst jaan, hè.
Ja. En ik haw, ik ha ek lêst fan diabetes. Kin it wêze dat de tennisearm dêr ferbân mei hâldt?

No, ik merk it net. Ik merk net dat dat yn 'e war is, mar ik tocht, no, je hearre wol faker minsken mei diabetes, dat dy, dat dy lêst krije fan 'e earms of fan 'e fuotten, dus bin ik toch bang.
Ja, mar dat binne faak dy lyts bloedfaatsjes, hè, wêr't se dan lêst fan krije. Dus uh, nee, dêr hat dit niks mei út te stean.

Dus dat kin ik wol fuort, fuortstreekje.

Oké, dat is noflik. Goed, no. En tinke jo, moat ik no foarearst myn rêst, myn earm wat mear rêst jaan? Of soe ik him eins earst wat mear bewege moatte júst? Tinke jo?
Nee, nee. No, dat is in hiele goeie fraach foar de fysioterapeut.

Hè, dus dêr soe ik toch even mei belje. Der binne wol ferskeidene hjir yn it doarp. Dus uh, sykje der ien út en meitsje even in ôfspraak mei ien fan hun en dan kin dy dêr, dy wol fierder mei helpe.
Oké, dan dogge we dat earst sa. En nachts, foar it koesen? Want ik koes dus min, omdat ik alle kearen, no, ik draai en wrot in soad yn myn sliep.
Ja, ja, dan wurdst der wekker fan. Dat snap ik, ja.
Ja, en dat is wol hiel ferfelend. Want ik merk, ja, ik draai eigentlik gjin hiele nachten. Gjin acht, acht, njoggen oeren yn 'e nacht sa't ik dy normaal altyd wol draai. Dus ik bin in hiel soad wurch ek oerdeis.

Kin ik dêr wat tsjin dwaan, om wol better te koesen? Of tinke jo, ik moat it der earst mar.

Probearje dat, helje it op. Begjin dermei, ôfspraak fysioterapeut.
Krij ik dêr, krij ik dêroer noch berjocht fan jim?

Oké, goed. No, gean ik dêr fan 'e middei nei ta, dan sjoch ik it even oan en as it mei tsien dagen net better is, dan belje ik wer even.
Ja, dan bellest even en dan planne we dy yn en dan moat dokter even nei dyn earm sjen.
Goed, dan dogge we it earst sa. Tige tank.
Ja hear, betterskip.